No, goeiemiddei dokter.
Goeiemiddei, hoe is it?
No, net sa bêst, oars hie ik hjir net sitten hjoed.
Nee, dat is wier. Wêr, wêrom binne jo hjir?
Ja, no, it giet eigentlik in bytsje om, om de. Ik haw lêst fan, ja, wat bûnzjende pineholle. It sit, ja, eins allinnich oan 'e rjochterkant. Uh, de pine is der net kontinu, mar as de pine der is, dan kin it wolris in hiele dei duorje. En dat is hiel ferfelend want dat, no, it beheint my yn myn funkjonearjen. Uh, ik kin net mear wurkje dan. Ik wurkje uh, op in kantoar, ik ha in kantoarbaan. Mar it slagget dan net mear om nei myn skermen te sjen. Uh, ik kin net oer fûl ljocht en ek net oer hurde, hurde. Ik fiel my der ek wolris wat mislik by, it is, ja, it komt echt op in punt dat as ik dy oanfallen ha, dat it sa dreech is, dat ik eigentlik gewoan hielendal niks mear kin útsein gewoan thús op bêd lizze yn 'e stilte en yn it tsjuster. Ja, it liedt ek wolris wat ta konsintraasjeproblemen. ja, it, ja, it is wol slim wurden. Ik woe wol graach witte wêr't ik lêst fan ha en dêrom tocht ik, ik kom even by jo op 'e praktyk.
Ja, dat is goed dat jo der binne. Uh, jo seine, oan 'e rjochterkant. Sit it dan ek mear oan 'e foarkant, achter it each? Of sit it mear oan 'e achterkant? Of?

De foarkant. Oké.
Mar net rjocht achter de eagen.
Net rjocht achter de eagen. Oké, nee, is goed. En jo seine fan ja, it wurdt steeds slimmer ek. Sinds wannear wurdt it slimmer.
No, it komt en giet. Uh, mar it is, ik ha al twa jier wol lêst fan 'e klachten mar de lêste trije moanne komme de, ja, komme de oanfallen wol hieltyd faker en heftiger foar.
En hoe faak komme de oanfallen foar?
No, ik soe sizze, ik ha soms wolris in dei fan net, mar seker wol trije, fjouwer kear yn 'e wike.
Trije, fjouwer kear yn 'e wike, en dan is it ek de hiele dei dat jo dan?
In oantal oeren.
In oantal oeren.
Ja, mar it is faak noch net moarns as ik opstean, mar dan komt it eins in bytsje yn 'e rin fan 'e dei, gean ik betiid op bêd, dan is de oare deis, wurd ik wekker, dus dan duorret it wol de rest fan 'e dei, mar dan gean ik ek earder op bêd sis mar.
Ja. En sis mar, as jo der dan lêst fan, fan ha, wat ha jo dan dy dei of de dagen dêrfoar dien?
Ja, ik merk wol dat ik uh, as ik dy jûns dêrfoar of yn it wykein dêrfoar, as ik dan in pear buorrels hân ha, dan wurdt it wol, dan is it altyd wol slimmer. Benammen op moandeis, dan ja, dan ha ik der wol gau lêst fan. Mar ik ha der ek wolris lêst fan as ik net in buorrel hân ha en ik, no, ik bin no ek in skoftke earst mar opholden mei drinken. Ik mei wol graach in bierke drinke, mar pineholle wurdt my te slim.
It is it net mear wurdich om in buorreltsje te drinken.
Nee, op it heden net, mar ik soe wol dêrnei wer werom wolle, want no ja, wat ik sei, ik mei wol graach in bierke.

No ja, wol in bytsje, want it beheint my no yn safier, dat ik uh, myn wurk net goed mear dwaan kin. No ja, en al it wurk dat ik op in dei net klear krij, dat, dat moat ik dan foarútskowe. Uh, en dat bout op en dat bout op en dat jout wol bulten ekstra stress foar myn gefoel. Mar ja, it moat wol gebeure want je witte op in gegeven momint ek net mear hoe lang, hoe lang't je wurkjouwer, myn baas, noch mei my meitinkt sis mar, no?
Ja. Ja, wol ferfelend. Hiel ferfelend dat jo dêr safolle lêst fan ha. Ja, dit klinkt wol echt as in klassike kasus fan migrêne. Ha jo dêr wolris fan heard?

Nee, dat is, migrêne kin wol hiel beperkend wêze en dat, no ja, wat jo sizze oer ik kin gjin ljocht mear ha, ik ha der de hiele dei lêst fan en ek wol meardere oanfallen yn 'e wike, uh, ja, dat is wol echt, dat klinkt wol echt as migrêne. En jo sizze ek al fan mear stress en mei in buorreltsje, dat jout it lichem, in buorreltsje jout it lichem ek al wat mear stress en dan wit it net mear sa goed wat it dermei moat en dan krije jo pineholle en dat is wol echt dy migrêne. En omdat jo ek sizze dat it oan ien kant sit, uh.
Ja, en hoe ûntstiet soks?
Uh, dat, no ja, hiel presys witte we it noch net. Uh, mar it is wierskynlik wol yts uh, neurologysk, dat jo, dat de faten dan wat, wat ticht begjinne te knipen, dat der dan wat te weinich.

Ja, yn 'e harsens, dat it krekt wat, krekt net helemaal lekker giet en dat je der dan de hiele dei noch, noch lêst fan ha. Uh, ja, ien fan de earste manieren om, om it tsjin te gean, is inderdaad stoppe mei drinken. No ja, dat ha jo al dien dus dat is in, dat is in hiele goeie, ferstannige keuze. Uh, en dêrneist, uh, neist stoppe mei drinken is ek de stressfermindering, is ek, is ek wol hiel belangryk. Uh, dus.

Hiel, ja, rêstich oan dwaan. Sjen oft jo mei jo baas yn oerlis kinne gean om miskien wat minder taken te dwaan of wat minder te wurkjen, sadat jo uh, yts mear oan je herstel fokusje kinne. En sadree't jo jo wer wat better fiele en wat minder lêst ha fan 'e migrênes, kinne jo miskien ek wol wer wat mear oppakke, want dan slagget dat ek wer.
Ja, want ik ha wol sa'n petear hân mei myn baas. Mar uh, ik kin my ek yntinke dat hy tinkt fan ja, mar hoe lang, hoe lang duorret soks? It kostet him natuerlik klauwen mei jild, as ik net produktyf bin. Uh, ja, hoe lang kin dit oanhâlde? Wurdt it groanysk of kin it wer fuortgean? Of hoe, hoe liket dat?
Meastal is it wol, no ja, chronisch fyn ik lêstich om dêrop ja te sizzen, mar by de measte minsken bliuwt it wol in lange tiid hingjen. Uh, en as jo dus wol minder stress ha en der is ek wol medikaasje foar, tsjin te jaan. Dêr ha we it sa noch even oer. Uh, mar hoe minder stress dat je krije, hoe minder faak dat jo in oanfal ha en hoe better jo jo dus ek fielen gean. Dus it is wichtich om dan earst it stressnivo wat te ferminderjen en dan langsumoan, langsum wer in bytsje op te bouwen, sadat jo ek wat mear ha kinne en jo ek langer better fiele. En dêr hat úteinlik jo baas ek in soad oan, want de mominten datst wol op it wurk bist, dan kinst wol goed, of yn ieder gefal better prestearje.
Ja, tinke jo, want ik ha dus in kantoarbaan, tinke jo dat, dat ik altyd nei in skerm sjoch, dat dat dermei te krijen hat?
Dat kin der wol mei te krijen ha, uh, as jo folle nei skermen sjogge, dat is in soad ljocht en dat, dat no ja, is net sa fantastysk foar de holle. Uh, dus it is ek wol, miskien handich om sa no en dan even, hiel even by it skerm wei te gean, dus as jo dan tweintich minuten oan it wurk west binne, even in minútsje in oare kant op sjen en dan wer oan it wurk te gean. Dat jout de eagen toch krekt even dat bytsje rêst wat se dan nedich ha, om dan wer fierder te gean.
Ja. En uh, jo seinen, der is ek medikaasje beskikber.
Ja, der is ek medikaasje beskikber. Uh, no ja, jo joegen al oan dat it meardere kearen per wike is, uh, dat jo der lêst fan ha. Dan komme jo yn 'e kategory chronische migrêne, dus net in akute migrêne wêrby oftst ien kear yn 'e safolle wiken in heftige oanfal hast, jo ha it wol faker. Uh, en dan kinne wy der, dan jouwe we faak wol medikaasje uh, no ja, om it toch te foarkommen dat jo yn in migrêne-oanfal komme. Uh, by de measte minsken wurket dat toch wol, dêr sil ik wol in resept foar foarskriuwe.

Uh, dêr ha we noch wer in oar medisyn foar. Uh, as jo, moatte jo ek spuie op it momint dat jo sa, mislik?
No, inkeldris.
Inkeldris? Oké. Dan sil ik jo twa dingen meijaan, uh, ien is in gewoan piltsje om te slikken. En as jo merke fan oh, dat kin ik echt net binnenhâlde, dan ha we dêr ek noch in setpil foar. Uh, dan kinne jo dy yn ieder gefal net útspuie.

Uh, dy skriuw ik beide wol, wol even foar. En as jo dan net mislik binne.

Ja, dat is sa.

Ja. En uh, ja, ik ha, ik haw ek net in hiel goed ritme merk ik. Uh, ik merk dat ik troch de wyks, dan moat ik altyd wol betiid, foar it wurk, mar yn it wykein, dan mei ik wol graach wat útsliepe en ek wolris wat letter op bêd. Uh, kin it helpe om in strakker ritme te hawwen? Of, of makket dat net in soad út?
Dat makket wol in, dat makket ek bêst wol in soad út. It, uh, jo moatte sowieso goed op jo, no ja, jo eigen sûnens lette. Dus ûnder oaren, wat jo ek al sizze, mei it sliepen, as jo dat gewoan standert op deselde tiid dogge en op standert deselde tiid wer út bêd, dan kin dat it ek al foarkomme mei, mei dy migrêne. Mar ek sûn ite, uh, no ja, jo soene al even stoppe mei de alkohol, dat is echt in, in superoplossing. En uh, ja, gewoan lette op jo sûnens. Dat is, dat is wol wichtich.
Ja, sa't ik sei dokter, ik mei wol graach in buorrel, of in bierke. Tinke jo dat dat yn 'e takomst wol wer kin? Of moat ik der no uh, definityf mei ophâlde? Want dat soe ik toch wol spitich fine.
Uh, ik soe no net sizze dat jo definityf stoppe moatte, mar we sille earst ris sjen oft it ek better wurdt mei, mei de migrêne-oanfallen. Mocht it no sa wêze dat jo aanst hast gjin migrêne-oanfallen mear ha, no ja, sowieso ha ik noait, ik jou noait it advys om te drinken, mar ik soe ek net sizze dan fan no ja, jo moatte it absolút net dwaan, want dat giet dan hiel slecht. Dat moatte jo sels ek in bytsje oanfiele.
Ja. Oké.
Want jo moatte ek in bytsje genietsje yn it libben.
Ja, ja, dat is it ek. No, it moat net sa wêze dat ik gjin wille mear ha yn it libben omdat ik altyd mei, mei pineholle op bêd lis.
Ja, dat is net, sa wolle we it net ha.
Ja, en ik bin, no, ik bin, fyn ik sels, wol in jongkeardel, ik bin twaëntritich. Is it normaal foar minsken fan myn leeftiid om dizze klachten te hawwen? Komt it in soad foar?
Sjochst it wol faker hear, de klachten. Minsken ha it der net sa hiel folle oer. Uh, mar it gebeurt wol geregeld dat ik minsken sjoch mei, mei migrêne-oanfallen. Jo binne absolút net de iennige hjir.
Nee. Oké. En wat binne no dan de eksakte ferfolchstappen? Jo jouwe my in medikaasje mei, en wat bart der dan?
Jo moatte alderearst sels lette op jo eigen sûnens, dat dat, dat jo dat gewoan, lekker op tiid op bêd, sûn ite, en uh, no ja, en foar de kommende tiid noch mar even gjin alkohol. Uh, ik jou jo medikaasje mei. Uh, tsjin de mislikheid en ek tsjin uh, tsjin de pineholle. En uh, ik tink dat dat it wol is sa'n bytsje.
Oké. En hoe lang moat ik it dan oansjen?
Uh, no, ik soe sizze, as jo oer, sille we oer trije maand wer even in ôfspraak dwaan? Sjen oft it dan uh, hoe't it dan rint. Mochten jo no tinke fan oh, it wurdt toch wol, it giet noch mear achterút, of ik ha der noch steeds hiel folle lêst fan en it wurdt mar net better, lûk dan even oan 'e bel en dan sjogge we wer.
Oké. Dus earst noch even trije moanne oansjen en as it tuskentroch minder wurdt, dan kin ik altyd oan 'e belle lûke.
Ja. Dat moatte jo altyd dwaan.
No goed, dan dogge we it earst sa. Uh, no, tankewol dokter.
Ja, gjin probleem.